No, suster, miskien kinst ris even sjen nei myn hannen. Want jo sjogge wol, ja, se stean wat bryk en ja, do witst, hè, ik ha in lyts túnke, en dêr mei ik stommegraach yn wurkje. Uh, ja, it is eins ek noch it iennige wat ik haw. Froeger hiene we in hiele grutte tún, toen ik noch, ja, mei de frou der noch wie. En uh, ja, ik wie altiten yn 'e tún beuzich. En uh, no, myn lust en myn leven. En uh, mar no de lêste tiid, ja, it giet steeds minder. Der binne fan dy lytse blomkes en eins moat ik dêr útbloeide blomkes úthelje. En uh, ja, dat, ja, dat docht in bytsje sear, it wol net mear en uh, ja, eins ha ik no al, no, miskien al wol in pear jier wat hurde stikjes sa yn 'e, yn. En uh, no ja, goed, dy sieten der. Ik hie der fierder ek gjin lêst fan, ik tink fan no, it sil wol. En uh, mar no, ja, de hannen fergroeie wat. It is uh, no, wat dikke, dikke knokkels krij ik en uh, se stean net mear rjocht. En uh, lêsten ek, no, wie ik oan 'e ôfwask, probearje ik in pantsje fêst te hâlden, en dy rûgelet my út 'e hannen en op 'e grûn en stikken. En uh, no, dat ha ik wol faker tsjintwurdich. En no ja, dus ik sit der wat mei fan ja, wat is dit? Wurdt it net erger hoopje ik, want dan kin ik miskien dat túnke überhaupt net mear ûnderhâlde. En uh, ja, kin ik ek mysels minder fersoargje, want ja, ik wol toch hiel graach wat op mysels bliuwe. Ja, binnen it hûs dan, mar goed, wol dat ik yn myn keamer bliuwe kin en sels dan de ôfwask doch en dat soart dingen. Dat uh, dus miskien kinne jo ris even sjen wat der oan 'e hân is.

No, sjoch, dat fan dy kromme hannen, dat spilet miskien in pear maand.

En se wurde wol steeds krommer, om it sa mar even te sizzen. It wurdt der net better op. Se fiele ek wol in bytsje stiif. En wat ik sei fan ja, ik wit net oft it dermei te meitsjen hat, mar dy, dy knobbels sis mar yn 'e hân, no, dy binne der al in oantal jierren. En dy wienen earst wat lyts en no, se wurde ris wat grutter en wat dikker ek en. Mar dat fan dat, ja, dy fingers dy't net mear meiwurkje wolle en dy't ek, no, ek wol wat pine dogge, ja, ik probearje dan sis mar ja, der wol trochhinne te gean, want ja, je wolle dingen dwaan, dus uh, en uh, en ja, soms giet it wat better dan de oare kear, mar as ik earlik wêze moat, dan is it sinds in pear maand, wurdt it der net better op.

En de minsken sizze ek fan no, it is in moaie tún. Dus no ja, ja, no't ik wat minder dwaan kin, ja, ik wie altyd dêr oan it snoeiskaren ek, mar ja, ik kin it hast net mear fêsthâlde.

Mar sa't ik, hè, sa jo belústerje eigentlik, spilet it bêst al in skoftke en miskien achterôf, hè, want ja, dat ha de measte minsken eigentlik. Hè, we gean mar troch, we gean mar troch.

Dus dat sil fêst by jo ek uh, sa wêze. Uh, hè, totdat jo, no ja, tinke fan hé, no krij ik toch eigentlik wat mear klachten yn 'e, yn 'e hannen. Hè, jo sjogge miskien bepaalde dingen uh, feroarjen. Uh, jo ha net uh, earder uh, hè, by de, hè, by de húsarts uh, foar dit soart klachten west? Omdat jo tochten fan ik, ja, dit is oars as oars?
No, ik ha eins noait gjin lêst hân fan, fan 'e hannen, fan, no, de fingers, net mei it wurkjen.

Yn dy sin, nee, dat is, no, altyd goed west sis mar. Ja, behalve in oantal jierren dus, ja, dat ik dy plakjes ha mar ja, dat hie yn dy sin net sa'n mar ik koe gewoan alles wol dwaan. Dus ik tink fan no ja, it sil wol goed wêze, dat uh. Se hienen earder by it âlder wurden, myn heit dy hie it froeger ek, ja, fan dy frjemde hannen. Hoe âlder er waard, hoe krommer se waarden en hoe dikker de gewrichten waarden. En uh, hè, dus ja, dan tinke jo op in gegeven momint ek fan oh, ik herken dat wol. En ik wit dat hy ek wol, toen wie der folgens my al wat in stik âlder as dat ik no bin, dat er ek sis mar problemen hie mei it fêsthâlden fan dingen en dat it ek steeds dreger gie. Dus uh.
Ja, sa't ik no eigentlik belústerje, hè, eigentlik, jo binne my krekt in slach foar, uh, hè, uh, kin it bêst wol erflik, familiêr sis mar wêze. Hè, omdat jo, hè, omdat jo heit froeger ek, hè, uh, dit soart klachten hie. Uh, goed, toen wienen jo miskien ek noch, hè, of uiteraard folle jonger. Ha jo toen ek fan jo heit of miskien jo mem toen heard fan goh, wat it miskien wêze koe? Of uh, hè?
Nee, nee, dat wie de tiid fan no ja, dat hearde by it âlder wurden.

En uh, no ja, salang't je noch wat dwaan kinne, dan wie it gjin probleem.

Ik wit wol dat fan dat er op in gegeven momint ek wol muoite hie dus mei, hy rookte ek wol, dat er wol muoite hie om de sigaar sis mar dan goed fêst te hâlden ofsa.

En uh, en dan waard ek gewoan sein fan ja, dat heart by it âlder wurden. En no ja.
Ja, sa giet it dan faak.
dan rommele it wer fierder. En uh, no.

En dan sjoch ik ek wol minsken wat, wat huppeljen en oare dingen dwaan. En ik tink fan no, miskien uh, miskien binne der wol wat oefeningen om dy fingers wer wat rjocht te krijen, om wat better gefoel te krijen sis mar yn 'e dingen dy't ik fêsthâld. Dat, ja.
Ik sil aanst even inderdaad nei jo hannen sjen. Hè, jo joegen krekt ek oan fan goh, jo heit hie no, hè, miskien ek fan dit soart klachten. Ik wit net, ha jo ek noch broers en susters dy't miskien ek uh, hè?

Hè, it hoecht, hè, jo ha dan in hoop yn 'e tún wurke, fine jo noch steeds leuk. Mar jo wurde natuerlik ek âlder. Uh, mar hè, dit soart klachten kinne ek komme by drok yn it húshâlden, uh, froulju kinne it by it wask útwringen, uh, hè, dêrom
Ja, ja, myn suster. Mar goed, dy is noch wat jonger. Uh, dêr ha ik it lêsten ek mei oer hân en dy sei fan no, ik ha ek wol wat, wat hurde stikjes sa yn 'e hân.

Dy stean noch rjocht en dy kinne alles dwaan. Mar se herkende wol wat fan hé, ja, dy hurde stikjes sis mar. En ik ha ek field en toen, ja, der sieten wat fan dy opbolde knobbeltsjes sis mar.

Dy't wat, no, wat stevich wienen. En uh, no, dat haw ik ek, ja, by my binne se wat grutter dan by har. Mar uh, ja, dus yn dy sin tink ik ja, se is, no fiif jier jonger as my. Dus uh.

No, júst fiif jier lyn toen hie ik, hie ik ek noch gewoane fingers. Dus yn dy sin. Uh, hè, dus ik tink wol dat it wol wat te meitsjen hat mei har hûd yn 'e famylje, hè, genetysk sis mar. Dat dat wol yts is fan no, dat sy en ús heit sis mar en ik tink dan ek fan ja, krije myn bern dat no ek? Uh, mar goed. Fan is dêr wat oan te dwaan? Mar dat is by alles de fraach noch, mar.

Want ik sit sa tusken, hè, jo meitsje wat beweging, dus tuskentroch ha ik ek wol eigentlik al wat nei jo hannen, hè, der sitte inderdaad wat ferkrommingen yn. Ik sjoch sels ek al wat, no ja, toch wol wat bultsjes. Hè, jo ha der pine oan. Yn 'e tuskentiid, ha jo ek alris uh, ek in aspiryntsje of miskien wol wat oars of in salfke derop smard? Hè, want faak binne de minsken sels alles wat oan it dokterjen.
Ik bin allinnich, dus ik ha der net safolle doel oer. En it wie ek net in punt sis mar wêr't ik sa mei siet, dat ik tocht fan der moat wat oan dien wurde. Ja, no't it sis mar problematysker wurdt, no ha ik wol muoite. Dat ik tink fan no, kin der yts wêze wêrtroch ik sis mar wer wat soepele fingers krij.

Dat ik dingen better fêsthâlde kin.

Mar de pine is wol, no, sis mar, draachlik?
Ja, ja, sjoch. Ja, wat is draachlik.
Ja, wat is draachlik.

En uh, ja, wat ik sei, fan, sûnder pine is it net.

Mar it is ek net sa dat ik uh, fan pine krimp of wat dan ek, omdat ik, no, dat net mear dwaan kin.

Mar ik sis ek altiten fan goh, hjoed-de-dei hoege je eigentlik, hè, gjin pine mear te lijen. Dus, hè, de, mei alle respekt, de âlderein wol faak net oan de aspirines. Uh, uh, natuerlik, hè, de dokter sil hjir ek nei sjen of de fysioterapy. Mar ik wol jo no eigentlik earst wol meijaan, hè, jo stean sowieso no al op foar zo nodig parasetamol.

Neame se dat. Uh.
En wat betsjut dat? Spegel?
Uh, ja, in spegel eigentlik, hè, yn it bloed. Dus stel, hè, jo meie dus, sa stiet it by ús yn it dossier, dat hie ik al sjoen, meie jo twa kear deis, hè, twa parasetamol ha.

Dan soe ik wol sizze fan goh, nim dat mar. Hè, uh, wannear ha jo bijvoorbeeld it meast lêst derfan? Is dat echt as jo noch wat yn 'e tún beuzich binne? Of moarns as jo de hiele nacht sliept ha?
Ja, moarns as ik sis mar út bêd kom, dan binne se stiif.

En dan uh, wurdt it wat soepeler.

Mar as ik dan sis mar bepaalde dingen doch, sa as yn 'e tún.

Uh, en sjoch, ja, parasetamol, ja, ik wit, der is wol faker tsjin my sein fan nim sa'n parasetamol. Mar ja, sa, ja, ik bin net sa, sa opfoed dat ik dat sis mar doch. Ik tink fan ja, as ik no, ja, hiel erge pine ha of, of ik bin hiel erch siik, ja, dan nim ik miskien in aspiryntsje.

Mar uh, foar de rest net samar.
It, it is uiteraard, hè, jo eigen keuze om se wol of net yn te nimmen.

Mar ik, ik ried it jo wol oan, hè, met name om earst moarns betiid, as jo fan bêd ôf komme, mei in stikje bôle of wat jo ite, om dan toch eigentlik de twa parasetamols yn te nimmen. Dan ha je de nacht sis mar hân, hè, jo sizze oh, it is wat stiif, stram.

Jo meie eventueel letter op 'e dei, hè, sa stiet it yn it dossier, hè, meie jo nochris in kear uh, twa ynnimme. Uh, dan soe ik dat bijvoorbeeld middeis fiif oere of jûns acht, njoggen oere foardat je wer op bêd gean, hè, en dat bedoelde ik krekt ek eigentlik, hè, doch dat earst ris in wike, tsien dagen lang. Dan bouwe jo in spegel op, hè, yn it bloed.

Wurde se ek dêrtroch wat soepeler? Want dat is ek wat ik sa graach wol, want dan kin ik ek wer dingen fêsthâlde, dingen better yn 'e tún dwaan.
Ik, ik soe foaral ek, ek sizze uh, uh, hè, fan, hè, jo binne noch, of wolle noch aktyf wat yn 'e tún, hè, foar safier't it mooglik is, is it wol goed om de fingers eigentlik sa folle mooglik uh, te bewegen. Dus net tinke fan oeh, ja, ik, ik moat toch mar in stik minder dwaan. It moat wol draachlik wêze. Mar miskien is it aanst mei de parasetamol wol wat uh, draachliker. Hè, uh, dan kinne we dat bijvoorbeeld earst tsien dagen útprobearje. Ik nim dan, hè, uiteraard dizze ynformaasje ek wer mei, want ik kin wol sizze ja, jo, hè, hè, jo jouwe oan fan goh, kin de fysioterapy ek wat foar my betekenje. Uh.

Uh, earlik sein, mar goed, tink ik net dat dat echt de oplossing, mar it kin wol in moai helpmiddel wêze, dat dy miskien krekt jo noch wat ja, tips en trúks jaan kin om miskien krekt wat oars te bewegen.

Uh, dat nim ik wol mei ek nei de húsarts, uh, hè, as dy seit, hè, dan kin dy waarskijnlik sizze fan goh, ik tink dat it foar jo wol ferstannich is om fysioterapy. Hè, dy kin dat dan sels eigentlik ek beoardielje.

Uh, no ja, en de húsarts, dy, hè, sil der sels uiteraard ek nei sjen. Uh, sels tink ik, uh, goed, hè, omdat ik natuerlik ek al jierren yn 'e ferpleging uh, sit. Uh, miskien ha jo ek wolris fan uh, hè, artroaze heard. Hè, dêr passe eigentlik de klachten wol wat by. Pynlik, stiifheid, wat, ja, ferfoarming uh, fan de fingers, hân.
Dus dan sit dat dan allinnich yn 'e hannen? Want ik tink dan fan hé, ik ha eins allinnich lêst fan 'e hannen en net fan 'e knibbels of oare gewrichten.
Nee, mar, hè, jo jouwe echt, hawwe it echt mear sis mar yn, yn, no ja, yn 'e hannen, yn, yn de fingers. In oar kin it yn 'e knibbel ha, dus it kin yn meardere gewrichten kin dat eigentlik foarkomme. Mar dat is by iderien ek wer ferskillend. Hè, ien dy't him.

Dus uh, ja, dat soe bêst kinne, dat dat, of ja, eigentlik wit ik dat hast wol seker, dat dat in grutte rol meispile hat.
Is it dan in soart slitaazje? Dat artroaze? Of?
Uh, ja, sa kinne je it eigentlik wol besjen en uh, uh, en slitaazje uh, ik wit net oft je dêr miskien krekt ek yts mear fan witte, we witte allegear wol dat slitaazje net uh, folle better wurde sil.

Hè, wy sizze dan ek en de húsarts sil dat ek beneame, uh, mocht dit der eventueel út komme, hè, miskien seit er ek fan goh, ik wol nochris even jo bloed ôfnimme. Hè, fan binne der mear ontstekingen oanwêzich, hè, yn it bloed kin we natuerlik ek in hoop sjen wat der wol en net oan 'e hân is. Uh, en dan komt dêr wat út, mei wat ik jo krekt al sei fan goh, begjin earst toch mar mei de parasetamol. Dat wol ik jo toch echt meijaan. Uh, en dan kinne we sjen oft dat miskien, hè, jo yts helpt en dat it yts draachliker wurdt. Uh, dan binne we wer in stikje fierder. Uh, ja, sa.